Ja, sinds in pear moannen ha ik oerdeis mar foaral ek nachts grutte toarst. En ik moat ek geregeld, faker dan oars, nei it húske.
Ja. En binne der mear dingen dy't jo.
Ja, ik ha it idee dat myn blaas faak sear docht en ik ha ek in pear kear in blaasûntstekking hân.

Oh, dêr freegje je my wat.
Want no sizze je fan, ik gean echt wol folle faker. Dus hoe faak gean je dan?

Ja, dêr kin ik ek net al te bêst fan sliepe.
Nee, dat snap ik wol. Dat snap ik wol. Ja. En jo sitte ek mei jo heup.
Ja en nachts toarst is ek hiel ferfelend. Dan ha ik in drûge tong.

Bedoele je licht yn 'e holle? Ja.
It liket my ferstannich, en toevallig ha ik it krekt mei, dat apparaatsje, om jo bloedsûker ris even te mjitten. En dat dogge we no, want no hawwe jo al iten. En dan kom ik moarnier betiid wer, want dan dogge we ek de nuchtere waarde. En nuchtere waarde betekent dat jo moatte wachtsje mei ite en drinke totdat ik bin west.
En hoelet komme jo dan ûngefear?

No, dat is moai op tiid.
En hawwe jo earder dat alris hân? De bloedsûker mjitte?
Nee, se hawwe noch noait de bloedsûker opnaam.
Dat giet mei in fingerprikje, mei in hiel lyts nuddeltsje, it fielt even net lekker mar it is sa wer foarby. En dan komt der in druppeltsje bloed en dat druppeltsje bloed dat doch ik op it apparaatsje, op it stripke, dat dogge we yn it apparaatsje en vervolgens mjit dit de bloedsûkerwaarde ôf. En foar jo is in normale waarde tusken de fjouwer en de tsien. En dan kinne we ek ris even sjen fan hoe sjocht dat der no út oer de dei. En dat soe bêst kinne te meitsjen hawwe mei de klachten dy't jo hjir nimme. En op basis fan dy waardes dan kin de húsarts en wy samen mei jo sjen fan wat soe jo kinne helpe om dêr wer in bytsje yn balâns te kommen. Want it klinkt oft dat it no net yn balâns is.
Nee, dat gefoel ha ik der sels ek by. Want ik bin ek faak wurch, sels as ik nachts goed sliept ha. Ik sjoch ek wolris wat wazich en ik fiel my ek wolris wat draaierich en ik ha ek wol lêst fan de fuotten.
Oh ja. En watfoar lêst hawwe jo dan fan de fuotten?
Ja, se swelle wat op. It fielt dan swier oan.

Nee, it is ek wolris wat gefoelleas.
Oh ja, ja presys, ja.

Ja. No, dat binne wol symptoamen dy't klinke as dat it past by mooglik sûkersykte, of wol diabetes.
Ja, fan diabetes hast ek noch type ien en type twa toch?

Kinne jo oanjaan wat it ferskil dêryn is?
Diabetes type ien hat faak in erflike oarsaak en diabetes type twa hat faak te meitsjen mei bijvoorbeeld leeftiid of leefstijl kin meispylje. En it is dus even sykje by jo fan hoe binne jo yn de waardes oer in dei hinne en binne oanpassingen yn de leefstijl foldoende, kinne we it dêrmei stjoere, of je gean ta nei wat ûndersteuning fan medisinen. En hoe't dat derútsjocht dat is echt afhankelijk fan hoe earnstich of net earnstich de situaasje is.
En hoe giet it oer it algemien by diabetes, is dat yts dat op in selde nivo kin bliuwe of is it yts dat altyd achterútgiet?
Stel dat jo, dat we it mei oare fieding, of oare leefstijl it goed yn balâns kinne bringe, en jo behâlde dy nije leefstijl, dan kinne jo dêr prima sa mei leve. Mar it kin ek wêze dat jo sa'n diabetestype hawwe dat jo in protte oan it skommeljen binne, yn dy waardes, en dan freget it soms medisinen. En dat is, dêr moatte je dan faak earst wol goed op ynsteld wêze. Dus dat duorret soms even foardat jo wer wat yn balâns binne en dan bliuwe jo ek afhankelijk fan dy medisinen.

Ja. Dêr begjinne we mei.